Hallo. Uh, ja, ik bin hjir eins want, nou, de ôfrûne ik tink trije moannen ha ik, ja, krij ik de hiele tiid hiel erch toarst. En ik tocht earst fan ja, it is simmer dus miskien wol ik dêrom mear wetter drinke, mar ik ha in hiel soad toarst, moat telkens nei de wc. Ik ha wierskynlik twa kear in blaasûntstekking hân, ik bin dêrfoar net nei de dokter west, uh, ja it bliuwt oanhâlden en myn blaas bliuwt ek sear dwaan, uh, en ja ik wit net wat it wêze kin.
Nee, no, en wêr tinkst oan? Oan sûkersykte?

Hast dêr wolris fan heard?
Nee, eigentlik net.
Nee. Ja, sûkersykte, dat soe wol kinne, want dêr liket it wol op. Hast ek in drûge mûle?

Want dat binne symptoamen derfoar, dus in drûge mûle en in protte drinke en altyd toarstich en wat ôffalle en o sa faak nei de wc, pisje. Dus dat soe samar kinne, dat dat it is. Mar dêrfoar soest dan nei de húsarts moatte, dan kinne se dus even in bloedtest dwaan en in urinetest, want yn dyn piswetter kinne se sjen oft der dus sûker yn sit, oftst sûkersykte hast. En yn dyn bloed kinst it ek sjen, in dripke bloed. Mar dat moat dus by de húsarts.
Uh, ja, mar kin dat? Want ja, ik ha myn dieet net oanpasse, ik yt gewoan trije dagen per dei, of trije kear per dei. Uh, en ik sport ien kear per wike, ik doch oan hurdrinnen, mar ik ha niks feroare de ôfrûne trije moannen, dus ik bin net, ja ik bin wol ôffallen, mar net dêrtroch. Hoe kin ik dan ôffalle?
Nee, mar, ja, dat heart toch by it syktebyld. Dat is de feroaring fan de alvleesklier en de eilandjes van Langerhans, dêr wurdt dus je ynsuline yn oanmakke en ja, as dat yn 'e war is troch ien of oare reden, dat kin ek troch fan alles wêze, mar dat kin dokter better fertelle, en dan kin it hiele systeem yn 'e war wêze yn it lichem. Dus der is fan alles te krijen en te keap. En ik kin dy in pedikuere of dêr ried yn jaan. Kinne myn klachten ek oergean? Want ik moat no konstant nei de wc, ik wurd nachts wekker, ik moat nei de wc, en dat is wol echt hiel ferfelend, dat dat de hiele tiid sa is. Ja, as it allegear yn kaart brocht is en it is op regel by de diabetesferpleechkundige, dan gean de klachten faak oer.

It kin troch medisinen, of troch in diëtiste.
Oh, dus ik moat op dieet?
Ja, it is faak net dieet, mar in oar leefpatroan. Se hjitte wol diëtiste, mar ik wol it persoanlik noait in dieet neame, want in dieet is faak tydlik en it is faak levenslang. Je moatte gewoan in bettere leefstyl oanpasse.
Oké, dus wat ik no doch, ien kear yn 'e wike sporte, is net foldoende?
No, dat is prima. Mar dat moatte je ek oan tiid ha. As je tiid ha, dan kin dat ek faker, mar bewege, dat bringt de sûkers nei beneden. Dus dan kinne je yn ferhâlding mear koalhydraten ite as jo genôch bewege. En as je net bewege, ja, dan fleane dy sûkers omheech. En dat kin skealik wêze foar jo organen.
Sûnt de basisskoalle wie ik altyd in bytsje oan de, ja, dikkere kant, krekt net oergewicht. En dat is eigentlik altyd sa bleaun. Mar is dat ek in reden dat ik dit no earder ha, of makket dat neat út?
Dat kin wol, je binne natuerlik ek al oer de sechstich, en minsken fan oer de sechstich, ja, dan rint de kâns, as je wat te swier binne, dan kinne je diabetes type twa krije.

Omdat jo fet opslein wurdt, en omdat jo mear fetsellen by jo ha, wurdt dat wer omset yn sûkers, as je se net brûke. En dat sweeft wer yn je bloedbaan en yn je lichem.
Soe der ek in oare oarsaak wêze kinne foar de diabetes?
Ja, diabetes is wol erflik. Dus dat soe kinne, as ien fan de âlders it hat, dan ha je wol wer mear kâns.
No, myn pake hat wol diabetes, mar myn mem net.
Dan rinne je wol wer in bytsje mear kâns. Mar je kinne der sels dus in hiel protte oan dwaan, as je dus wat oan je gewicht dogge en wat sûner leve, dan kinne je dy sûkers in hiel ein wer werom bringe en dan kinne je it sels safier rêde dat je net afhankelijk binne fan ynsuline, mar allinnich fan in tabletsje, of sels helemaal sûnder kinne. Mar dat moat in diabetesferpleechkundige mei jo besprekke.

Der is in diabetesferiening, dêr't je lid fan wurde kinne, en dêr kinne je ek in hiele protte fine, hoe't je leve moatte. En dêr kinne je earst ek noch in hiele hoop mei foarút.

Alle sporten kinne yn prinsipe. Alle sporten, as it mar beweecht, mar swimme is hiel goed.
Oh, en wêrom is swimme dan hiel goed?
No, omdat je dan alle spieren brûke en gewichtsleas binne yn it wetter.

Ja, dus, as ik no gewoan goed begjin mei bewege, dan kin it noch sa wêze dat ik net fierdergean dan de pre-fase?

It is omkearber, seker, mar hoe gauer as jo dêryn foarsjogge, hoe better natuerlik.
Ja, want ik ha no trije moannen lêst, is dat al te let, as ik no nei jo ta gean? Of is dit noch in goede tiid?
No, it is seker tiid dat je nei in spesjalist gean derfoar.
Uh, ik wurd ek, ik sliep dan in hiele nacht, ik sliep gewoan goed, en ik wurd dan hiel wurch wekker. En as ik dan soms opstean, dan wurd ik yn ien kear wat swart foar myn eagen en dan wurd ik hiel duzelich. Komt dat ek troch diabetes?
Ja, dat kin wêze, dat je ynienen wer hiele lege sûkers ha, want jo sûker is net op peil, dus dat wol net sizze dat jo fierste heech binne, mar jo kinne ek fierste leech wêze. No, en dan wurde je duzelich.
En kin ik dan ek gewoan wat sûker nimme?
Dan moatte je ite. Ja, ite, en yn beweging, en dan komt it wer op peil. Mar ik soe yn alle gefallen nei in húsarts gean en sa gau mooglik je urine teste litte en bloed, sadat it yn alle gefallen yn kaart komt wat der oan 'e hân is.